No, Geartsje. Is it goed dat ik Geartsje sis, mefrou De Vries? Ja?
Ja, dat is helemaal
Bêst, ja. Uh, ik hie trochkrigen dat jo weromkaam binne fanút it sikehûs mei diabetes type twa. En dat is wêrom't ik, ja, fan 'e middei by jo bin.

Myn frou en ik meitsje ús ek wol wat soargen, hè, oer wat der giet gebeuren en oft ik medisinen brûke moat en, dus ja. Dus ik fyn it allegear hiel spannend.
Ja, dat kin ik begripe, ja. Miskien wolle jo ris begjinne mei te fertellen wêr't je tsjinoan rûnen? Welke klachten jo hienen?
Uh, no ja, it binne in bytsje fage klachten. Uh, en ik hie it ek net echt hiel gau yn 'e gaten, mar ik wie, ja, hiel faak wurch. Sels as ik gewoan goed sliepte en ek nei fakânsjes ensa, ik bleau mar wurch.

En uh, ja, as ik, as ik soms wat woe lêze, dan draaide it wat foar myn eagen en in bytsje wazich en ek as ik dan opstie, dan tocht ik pfoe, ik fiel my net helemaal goed. Uh, ja, ik hie ek folle toarst. En no ja, dus dan gean je ekstra drinken en ek nachts wol en oerdei en no ja, dan gie ik ek wol faker nei de wc.

Dus ek dat wie dat net echt, dus eigentlik alles uh, ja, by elkoar. En op in gegeven momint in pear kear blaasontsteking hân, no ja, en dan tinke je ek no ja, dat komt ek troch dy toarstichheid ensa. Wat is der no oan 'e hân?
Ja, drink ik wol genôch miskien?

En ek wol gewoan wetter, mar nee, it holp eigentlik niks.
Nee, nee. Nee, en wat tochten je doe?

Ja, ja. En jo partner, wat fûn dy derfan? Want dy hat it ek wol fernaam tink ik?
No ja, dy sei op in gegeven momint wol fan moatst miskien toch mar ris even nei de húsarts, want foar dy blaas hie ik wolris by de húsarts west, mar goed, dan krije jo wat antybioatika en dan gie it ek wol wer better. Uh, dus dy sei wol op in gegeven momint fan uh no, Geartsje, do moast eigentlik wol even opnij nei de húsarts. En no ja, dat ha ik toen in tiidsje noch tsjinholden, ik tink no, it wurdt fêst wol better. We wiene op fakânsje en uh, mar it waard net better, dus toen bin ik toch mar even nei de húsarts west.

Ja, ja, dus dêr skrok ik wol fan, dat dy sei fan ja, dit, ja, moatte we toch mar even fierder ûndersykje wat der oan 'e hân is.

Uh, no, folgens my hat hy my toen drekst wol trochstjoerd nei it sikehûs.

Binnenstebûten keard. Ja.
Binnenstebûten keard, it bloed, de eagen, op 'e weechskaal. Ik waard helemaal ûndersocht.
Ja. En watfoar gefoel joech jo dat? Wiene jo dêr tefreden oer? Of is it ek wol eangstich?

Ja. En doe krigen jo de útslach, doe wie it diabetes type twa.

Dus it komt ek wol yn 'e famylje foar.

Mar ja, dat wie froeger, hè, dus dan, ja, ik wit wol, dy moast op in gegeven momint ek prikke. En no ja, dat wie allegear net sa leuk en op in gegeven momint noch in foet derôf en uh, dus ja, ik skrok der wol fan. Ik tink ja, dat hoech ik net te hawwen natuerlik.
Dat wol ik net ha, nee.

Myn pake, en ja, de sus fan myn pake eigentlik ek. Dus uh, ja, oan myn, oan myn memmeskant komt it wol foar. Mar myn mem dan wer net, mar myn pake wol, ja.

Mar dy wie ek wol grou, hear.
Ja. Ja. No ja, dat kin. Want hoe sit it mei jo gewicht? Want uh, even sjen, yn 'e oerdracht seach ik dat jo wat ôffallen wienen de lêste skoft?
Ja, dus dat wie ik eigentlik wol blij mei, want ik bin eigentlik ek wol wat te swier.

Ik ha ek wol, no, net te folle hear, ik yt fierder ek wol gesond fyn ik sels, mar uh, ja, ik bin eigentlik wol krekt wat te swier.
Ja, ja. En wat ite jo sa al? Want iten, we hawwe it der no toch oer, mar hoe sjocht jo ytpatroan derút op in dei?
No, moarns twa stikjes bôle. Wat sjem derop. Uh, in bekerke molke, kopke kofje. Ja, ik ha dan wol sûker yn 'e kofje.

No ja, dan om in oere of tsien, dan drinke we wer in kopke kofje en dan dogge we der faak wol wat lekkers by.
Ja, en watfoar soart lekkers is dat?

Ja, wy hâlde wol fan wat, we passe op ús goed tuskentroch.

Griente, stikje fleis, lekker sjú derby. En dan in toetsje. Faak ek wol yts swiets.

No ja, en dan middeis uh, no ja, wat fruit faak. Ien, twa stikken. En dan jûns ite we, ite we wer bôle.
Ja. No. Klinkt yn ieder gefal wol as in goede maaltyd sa. Ja. Want hie, hie it sikehûs jo ek noch trochstjoerd nei in diëtiste of ha jo dêr noch in ferwizing foar krigen?
Uh, no, se ha wol sein dat dat wol ferstannich wie, mar dat ik dat mar even mei jo beprate moast.
Ja, bêst, ja. Ja. Nee, want hè, jo hiene it oer jo pake en jo sus hiene it, hè, want sakrekt seine jo ek fan no ja, hè, hoe kom ik deroan? Of hè, wêr komt dit wei? No ja, it kin natuerlik dat it erflik belêste is, hè, dus dat it yn 'e famylje faker foarkomt. Froeger wie type twa wie wol âlderdomsdiabetes, hè, dus dat it yn 'e famylje faker foarkomt. Froeger wie type twa wie wol âlderdomsdiabetes, hè, dus it liket der ek op datst it pas krijst ast âlder bist. No, jo binne achtenfyftich dus sa âld is dat noch net. En tsjintwurdich is it, wurdt it folle mear linkt oan overgewicht en leeftstyl. Hè, dus hoe't je yn it leven stean en wat je allegear ite en oft je in protte bewege en dat soart dingen. Dus uh, it hoecht net echt genetysk te wêzen. Hè, dus dêrom frege ik even wat útgebreid ek nei it iten en ek nei dy diëtist om even te hearren fan no, ja, watfoar ynformaasje ha jo dêr al oer en hoe, hè, wêr binne jo mei dwaande. Want ja, as jo nei jo pake sjogge, watfoar iten hie hy? Spesjaal iten, of iet hy alles wat der mar wie, of?

Ja, en ik hâld ek net fan dat folkoaren ensa. Dus foar, ja, foaral wyt fyn ik hiel lekker.

En uh, ja, ja, ik ha ek wolris wat fleis ensa op 'e bôle, mar it leafst is it wol mei roombûter en hagelslag.

En sjem. Sjem fyn ik ek hiel lekker. Ja.

No, ik bin net echt in sporter, nee.

Nee. Ja, ik, we ha in hûntsje dus ik rin wolris in stikje. Ik lit him even hjir foar de doar út, mar uh, nee, ik bin, froeger wol, froeger ha ik wol sporten, dan follybalde ik wol. Mar uh, nee, sûnt in jier of tweintich, eigentlik sinds dat tweintich, tritich, dat de bern der wienen, bin ik net mear te sporten west.
Is it der net mear fan kaam.

No, eigentlik itselde. Nee, ja, dy sport eigentlik ek net, nee. Dy, nee, we fine it gewoan gesellich yn 'e hûs en in bytsje bûten yn 'e sinne sitte, dat is prima, mar in stikje rinne, dat noch wol. Mar we moatte net bûten adem reitsje.
Nee, nee, it is net hiel, jim sitte net op in feriening om te sporten sis mar?

Nee, moai. Want dy diëtist kin dêr folle mear oer fertelle, hè, mar as ik jo iten, hè, hear wat jo sa ite, dan sjocht dat der op sich net ferkeard út hear, want wat jo ite, dat is wol normaal, hè, wat in bytsje yn de schijf van vijf past. Uh, allinnich ja, hè, ik wit net oft dy sjem bijvoorbeeld, hè, oft dat bijvoorbeeld halve sjem is, hè, oft dat dat.

Oft it minder sûker hat. En sjoch, wat lekkers en sûker yn 'e kofje, no ja, dêr soe noch wol wat winst te beheljen wêze hè, as jo sizze fan goh, hè, wat soe ik feroarje moatte. No, ik kin net sizze dat folkoaren bôle drekst better is, hè, mar ja, fezels brekke wat langsumer ôf yn it lichem, dus hat it lichem der wat langer plezier fan. En alles wat je, wat snelle sûkers hat, sa as sûker yn 'e kofje of uh, sjem, hè, wêr't in protte sûker yn sit, dat uh, ja, dat jout in pyk, hè, yn sis mar de sûker en dan sakket it hiel snel wer fuort. En as jo bijvoorbeeld folkoaren bôle ite, dan sille jo sjen dat dat langer duorret foardat it lichem dêr klear mei is en ha jo ek sneller en langer in sêd gefoel en dan ha jo net sa snel sin yn even wer wat oars. Hè, dus dêr sit wol wat dingen yn dy't eventueel feroare wurde kinne. Uh, mar ja, it moat natuerlik ek net in gevangenisrezjym wurde wêr't jo sizze fan oh, mar ik moat en oeh. It moat ek leefber wêze, hè, dus dêr soe, dêr soenen we nei sjen kinne. Uh, út ûnderfining wit ik dat in diëtiste eigentlik folle mear wat oer fertelle kin. Sjoch, de kaloryen, dat makket natuerlik wol ferskil yn, as jo wat, wat dikker binne of dat jo wat. Binne, mar as ik it sa hiel snel sjoch tink ik no, dit sjocht der net hiel kaloryfol út, dus dat sil wol in bytsje tafalle. mar dan soene we it ris trochrekkenje moatte. Uh, en bewege, sjoch, it is net per se nedich om bot te sporten bijvoorbeeld, hè, want dan binne je eigentlik hiel aktyf en lang. Mar bijvoorbeeld kuierje soe ek al wêze, hè. dus as jo in heal oere kuierje op in dei, is ek al hiel goed yn it sporten. Dus ek dêryn soene we even sjen moatte fan wat jout dat no en wat past by jo, hè, en by de partner. En wêr gean we dy grins oer. Mar goed, dêr kinne we yn in folgjend petear ek noch wolris wat fierder nei sjen. Hè, mar bewege jout ek foar de spijsvertering, hè, jout dat it verteren fan it iten wat makliker giet. Uh, soarget der ek foar dat, ja, it gewicht wat stabyl bliuwt en dat wurket allegear mei oan it better kontrôle hâlden fan de symptoamen fan de diabetes.

Ja, ja. En hat it sikehûs dêr al wat fan sein, fan 'e fuotten? Want dat ha se ek ûndersocht nim ik oan.
Ja, en se binne wat opswollen en dêrtroch sitte de skuon net altyd even lekker en dan foaral yn 'e rin fan 'e dei, dan, no ja, dan sette se toch wol wat op.

En uh, ja, ik bin ek wol bang, want ik ha ek in bytsje op ynternet sjoen fan hè, fan wondjes en fan dy nagels ensa, dat ik dêr wol foarsichtich mei dwaan moat. Mar uh, ja, dus dat helpt ek net om einen te rinnen, want dat, ja, is wol in bytsje ferfelend.
Dat fielt ek oars mei dikkere fuotten as dat gewoan is, ja. ja. Is, ja. ja, oké, ja. uh, it is. Uh, it is natuerlik sa dat uh, as jo yn beweging binne, hè, dan helpt sis mar de spieren helpe derfoar dat it focht wer út 'e fuotten komt, hè. En focht komt dan eigentlik út de bloedbaan en dat soe wer werom moatte nei it hert. En as je wat mear stilsitte, dan kin dat eins wat, ja, wat yn 'e fuotten achterbliuwe sis mar. En troch yn beweging te kommen, dan stimulearje dy spieren de bloedfaten om it wer nei it hert ta te pompen sis mar. Mar. dus ek dêrfoar jildt dat mear bewege eigentlik wol wat better wêze soe. Mar ha se ek in test dien by jo foar it gefoel yn 'e fuotten bijvoorbeeld?
Ja, folgens my wol. Folgens my ha se dat wol dien.
Faak mei sa'n hiel lyts kwastje sis mar, dat se even sjogge oft jo it noch fiele. Ja.
Ja, ja. Ja, ik fielde it noch wol, ja.
Oké, bêst. Hè, want no ja, ien fan de uh, klachten dy't op termyn ûntstean kinne, is neuropaty, ik wit net oft jo dêr wolris fan heard hawwe?
Nee, ha ik noch noait fan heard.
No, dat is zenuwschade dy't seker oan 'e fuotten ûntstean kin, wat derfoar soargje kin dat it gefoel út 'e fuotten wat fuortgiet. No, en eigentlik sakrekt seine jo oer wûntsjes ensa, no ja, ik hear wol, jo binne der alert op, hè, dus jo sjogge dêrnei. Mar as jo neuropaty ha, dan fiele jo it ek net en as jo it net fiele, no ja, dan ha jo der lang sa snel net erch yn, en dan binne jo ek soms te let. Hè, mar goed, dêr is by jo gjin sprake fan, want jo fiele dat noch prima, dus dat is allegear noch hiel goed.

Nee, it hinget soms ek fan de fergoeding ôf. Meastentiids wurdt dat net fergoede, want it moat yn in bepaalde kategory falle, no, dêr falle jo net ûnder, want dêr binne de klachten net swier genôch foar. Uh, as jo al nei in pedikuere ta wolle, dan soene jo eigentlik ien útsykje moatte dy't it sertifikaat diabetesvoeten hat. Want dy binne dan echt spesjalisearre yn it behanneljen fan nagels, hè, mei minsken mei diabetes.

Mar it beskermt wol, allinnich ja.
Moat ik it sels betelje. No, ik tink, ik kin dat wol betelje dus ik tink dat ik dat dan toch graach wol.
Sjoch, jo soene ek in pear kear hinne gean kinne en sjen fan hé, wêr moat ik om tinke? Hè, en kin ik it dan sels? Hè, guon knippe it miskien te djip ôf of hè, moat ik se rjocht ôfknippe en dat soart trúks.

Ja. Ja, en no hie ik fan dokter hie ik no wat piltsjes krigen en dy moat ik slikke, mar uh, ja, wannear moat ik dy piltsjes nimme? En uh, moat ik ek noch spuitsje? Want dat hearre je toch ek wol faak
Ja, no, meastentiids is it sa dat as jo krekt start binne as diabeet mei type twa, dan krije jo metformine yn 'e measte gefallen. Uh, ien of twa kear deis, kin sels trije kear deis, no, en it hinget der in bytsje fan ôf. Ik wit net, ien of twa kear deis, wat sei de dokter?
Ja, twa kear deis moat ik wol in piltsje nimme, ja.
Twa kear deis, ja. Ja, dan is it moarns, hè, by it iten in tablet en dan jûns by de, by de maaltyd, ja, hoe hjit dat noch wer, bôle, ja. En let en dy kinne jo gewoan, kinne jo nimme. Ik wit net oft de húsarts ek noch cholesterolverlagende tabletten foarskreaun hat? Want dat is eigentlik ek wol standert, dat by dy metformine der ek noch statines foarskreaun wurde.
Oh ja, ja, dat wit ik sa net, mar dat soe, ik ha wol ferskillende piltsjes, ja.

Ja, dus dat hat kâns dat sis mar dêrtroch de bloedfaten wat tichtslibbe. Uh, en dat moatte jo foarkomme en mei diabetes ha jo wat in grutter risiko op golesterolferheging en it tichtslibben fan de ieren sis mar. En ja, dan is it ek wer mei it iten altyd even goed om nei te sjen, want dat soe mei in diëtiste noch altyd even goed troch te nimmen wêze, hè, want ik hear jo sizzen roomboter, no ja, wat dat betreft sil dat net de bêste kar wêze. Mar goed, dat kin sy better fertelle. Hè, mar, dy statines helpe der dan foar, hè, dy medisinen helpe der dan foar dat it bloed eigentlik better, dat it bloed, hè, dat it net klonterje kin.
Ja, ja. En as ik no toch sis fan hè, ik wol toch tsien kilo kwyt ofsa. Kin ik dan ek gewoan dan mei in dieet begjinne?
Ja, mar dat soe ik dan wol yn oerlis dwaan mei de diëtiste. Hè wat moatte je dan ite. En dan is it in kwestje fan útsjen fan ja, dan sille je gewicht kwytreitsje. Want as jo bijvoorbeeld de sûkerlatte stean litte soene, sille jo fernimme dat nei in pear wike jo al wat kwytreitsje.
Ja, ik bin eigentlik mear fan de crashdiets.
Ja, ja. Ja, in crashdieet seit it al, hè, crash ik stoart even del en dan kom ik der wer bovenop. En faak is it dêrnei wer sa't it wie. En eigentlik is it sa mei diabetes, as jo it folhâlde, hè, ja, dan sille de symptoamen ek safolle mooglik ferdwine. Want ik begriep dat der ek wat fragen wienen oer fan oft it, uh, groanysk wie of net? Type twa giet eins noait oer, allinnich it kin wol sa wêze dat de symptoamen tydlik ferdwine, en dan neame we it dat it yn in remize sit sis mar. En dat hâldt yn dat de klachten eins fuort binne, mar dat je it yn prinsipe noch wol ha. En as jo dan in crashdieet ha, stel dat jo dan sizze fan no, ik begjin wer alles te iten wat ik mar lekker fyn, dan kin it wêze dat ek de symptoamen en de klachten wer werom komme. Hè, dus dêr hat ek in dieet en in leefpatroan wol mei te krijen. Dus hoe mear jo dat folhâlde kinne, hoe better it is.

Ja, as je wat mear bewege, wat mear sporte, miskien wat, hè, krekt wat oare keuzes meitsje yn it iten, dan kin it wêze dat jo wat gewicht kwytreitsje en dat dêrtroch de klachten eins al foar in grut part ferdwine kinne. No ja, en dan ha jo dy klachten fan wazich sjen, vermoeidheid en al dat soart dingen, dy sille jo dan foar in grut part kwyt wêze. No ja, dan is it altyd sjen, hè, want ik sei it sakrekt al fan ja, wat past by jo. Ja, dat is natuerlik ek wêr't in bytsje de grins leit, hè, want as wy sizze fan dit moatte jo dwaan, mar jo sizze fan no, mar dêr stean ik helemaal net achter, dan wurdt it ek lêstich om dat fol te hâlden. Hè, en as we dêr in bytsje nei sjogge fan wat soe foar jo haalbaar wêze, no ja, dan kinne je altyd sjen fan hé, hè, hoefolle tiid ha ik dan nedich om dêr bijvoorbeeld oan te wennen of dêr in ûnderdiel fan myn leven te meitsjen.
Ja, en as ik no toch neist dat rinnen wat oars dwaan wol, wat is dan in goede sport dy't ik dwaan kin?
No, dat hinget derfan ôf wat jo leuk fine, ja.
Mar bijvoorbeeld swimme?
No, jo seine sakrekt follybal bijvoorbeeld, no, dat soe natuerlik ek kinne.

Dat is, no, froeger ha ik in protte oan follybal dien, no, uh, dat kin natuerlik ek op in rekreatyf nivo ek wêze. Hè, datst seist fan no, ik sykje hjir yn 'e omjouwing, ik sykje in klup, hè, miskien ek fan froulju fan deselde leeftiid dy't sizze no, dat is ek wol gesellich. En dan binne je toch yn beweging en dan hoecht it net op in topsportnivo, mar dan is it wol lekker om yn beweging te wêzen.

Hè, mar it is net sa dat de iene sport better is as de oare sport, dat makket net safolle út. It is eigentlik mear ek dêr wer fan wat past by jo, kin ik dat folhâlde, fyn ik it leuk, hè. Hè, want as jo sizze, uh, ik fyn it lekker om even wat lekkers by de kofje te iten. No, dat kin, hè, allinnich ja, wol realisearje dat dat natuerlik uh, altyd wol effekt hat op jo leefstyl.
Ja.
Hè, dus it is net sa mear as froeger, want jo pake, dêrom frege ik der sakrekt even nei, hè, dy moast miskien wol hiel strang, dy mocht hielendal gjin sûker mear ha. No, tsjintwurdich is it folle mear, no, yn prinsipe kin sûker wol, allinnich uh, ja, mear of minder jout ek minder, mear of minder medisinen bijvoorbeeld.

En hat ek wer effekt foar de langere termyn.
Ja. En as ik no dy medisinen, hè, jo seinen dan moarns en jûns.

Uh, stel no dat ik op fakânsje wol ofsa, dan kin dat ek gewoan?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

Mar dat giet wol wer oer?

Hè, en dit is wol it moaiste tablet wat der is. It bestiet no in pear jier tocht ik en dêrfoar hiene se hiele oare tabletten. En dizze soarget der eins foar dat jo lichemssellen eins hiel maklik opnimme kinne.
Ja, ja.
Want witte jo, wat, diabetes type twa presys wat der gebeurt yn jo lichem?
Nee, eigentlik net.

As jo, uh, as jo ite, hè, jo verteren dat sis mar, dan wurdt it yn lytse stikjes út elkoar helle. En dy lytse stikjes, dat is allegear brânstof foar it lichem. Hè, en de sellen yn in lichem, dy moatte ferbrâne en de sûkers, hè, koalhydraten, hè, dy wurde, hè, lyts makke tot glukoazemolekulen en dy moatte yn dy sellen komme, want dan kinne se ferbrâne en dan kinne se enerzjy leverje en dan kinne se dwaan wat se dwaan moatte.

En dan ha we twa soarten. Diabetes type één, no, dat hâldt yn dat de alfleisklier, it orgaan dat de ynsuline makket, eigentlik hielendal gjin ynsuline mear oanmakket. Dus dan ha je it net, no, dan moatte je spuitsje.

Mar dat is by jo net it gefal, jo ha type twa. En dat hâldt yn dat jo lichemssellen eigentlik net herkenne, jo ynsuline net herkenne en dus net sizze fan dy glukoaze mei nei binnen ta. No, dat helpt dy metformine, helpt derby en dy soarget derfoar dat dy sel de glukoaze opnimme kin.

Nee, eins net.

Nee. Soms is it ek gewoan pech of miskien toch in bytsje erflikheid, omdat jo sizze, jo pake en syn sus hiene ek diabetes. Dan kin it wêze dat, no, dat it toch in bytsje erflik belast is, dat kin. Ja.
Ja. En foar myn bern, kin ik dy noch yts meijaan?
Nee, yn prinsipe net. Eins itselde wêr't we it no steeds oer ha, hè, dus ja, leefstyl en wat ite je. No ja, dêr, ast dêrom tinkst, wurdt de kâns datst it krijst yn ieder gefal lytser.

Want dat is net sa.
It kin noch steeds komme.

En as, hè, stel no, dat it op in gegeven momint toch minder wurdt en ik moat spuitsje en uh, ha jo ienich idee op welke termyn dat dan gebeure kin? Of uh?
No, meastentiids is it sa dat dat, no, dat dêr wol tsien, tweintich jier tusken sit. Sjoch, it lichem kin yn earste ynstânsje mei dy metformine dy't jo krije, hè, kin it lichem sich goed rêde. As jo jo hâlde oan leefstyl en hè, miskien it iten wat oanpasse, uh, dan tink ik dat dat pas folle letter komt. En wat se dan spuitsje, we ha it noch net oer ynsuline hân, mar ynsuline is yn twa soarten, kortdurende en langwerkende ynsuline. Koart is, hè, as ik no ite soe, dan soe ik ynsuline spuitsje moatte, want oars kin ik it net opnimme. En langwerkend, dy soarget derfoar dat eins de hiele dei der in bytsje ynsuline is.

En dy lêste, dy wurdt by type twa ek wol brûkt.
En dat binne dy dinkjes dy'tst dan ek ûnder de uh.
Nee, dat is om te scannen oft, hoe't it mei de bloedsûker is.
Oh. Dat is, dat jout niks oan.
Nee. As it goed is, yn it sikehûs, hè, is jo bloed ûndersocht. En se seinen fan no, wat jo sûker is. As jo krekt iten ha nei in healjier, healoere, oardel oere, tot oardel oere nei dy tiid, dan stiicht de sûker. Hè, dus dan wurdt jo bloedsûker heger. Dan komt der ynsuline yn it lichem, fanút de alfleisklier, en dy soarget derfoar dat it sûker wer út it bloed komt en nei de sellen ta giet. En as jo diabetes ha, giet dat wat stroefer. By type twa omdat de sellen it net mear goed herkenne en by type ien omdat der gjin ynsuline is.

En dat wat jo beskriuwe, dy freestyle libre op de earm, dy soarget derfoar dat jo sizze kinne fan oké, wat is no myn bloedsûker. Froeger moasten se prikke, ik wit net, miskien die pake dat ek noch wol. Yn syn finger prikke. Mar goed, ast dat fjouwer, fiif kear op in dei dwaan moatst, dan wurde dyn fingers ek wat gefoelich, dat is ek net sa leuk.

Ja. Oh, dat is wol.
Mar dat, dêr binne jo noch lang net oan ta.

Jo binne krekt begûn, hè, dus it is, it is ek even sjen fan wêr, no ja, wêr kinne jo mei út 'e fuotten. Ja.
Ja.

Of moat ik dat helemaal allinnich regelje?
Ja. Nee, no ja, wy kinne jo dêryn stypje. De measte minsken kinne sich selsstannich wol spuitsje, allinnich, ja, moatte je natuerlik wol even witte wêr't je dan rekken mei hâlde moatte. Hè, dus uh, wêr moat ik dan spuitsje? Uh, wêr moat ik materiaal bewarje? Wêr moat de ynsuline lizze? En al dat soart dingen, dêr kinne we jo wol in skoftke by begeliede, totdat jo it selsstannich dwaan kinne.

No ja, sjoch, der binne natuerlik genôch minsken dy't miskien sichsels net doarre te spuitsjen, dan docht de partner dat. No, dat kin. Uh, mar as we it hawwe oer leefstyl bijvoorbeeld, en bewege. Jo seinen al, no ja, hè, wy binne wol in bytsje itselde.

Mar ja, it soe natuerlik wol gewoan fijn wêze as dyn partner dy dêr wat yn ûndersteune kin. Hè, dus wat seist fan oh, ik moat allinnich in blokje om, dat is natuerlik lang sa leuk net as datst seist fan hé, we dogge tegearre even in blokje om, hè. Dus tegearre wat aktiver, dus it stypjen dêryn, dat soe natuerlik al moai wêze. En it jildt natuerlik foar itselde foar it iten. Hè, ik sis net dat it drastysk feroarje moat, mar as der wat yn feroaret, no ja, hè, wat hâldt dat dan ek yn foar dyn partner en foar dyn bern?

Ja, ja, want ik wol eigentlik wol hiel âld wurde. Ha jo dan noch tips foar my? wêr't we it krekt hiel folle oer hiene.
It soe moai wêze as ik no sizze koe fan as je dit en dit dogge, dan kinne je hiel âld wurde, ja. Nee, it ienige wat, it sit toch altyd op leefstyl en op uh, uh, op keuzes dy'tst makkest mei iten en dat soart dingen, mar dat is noch steeds gjin garânsje datst lang of âld wurde soest. Dus der binne genôch minsken dy't wat foarser binne, dy't njoggentich wurde, en der binne minsken dy't slank binne en dy't by de fjirtich al ophâlde. Dus dat is net te sizzen. Dus it iennichste dat jo dwaan kinne, is soargje dat de klachten der safolle mooglik net mear binne. Hè, want dêr ha jo op dit stuit, ha jo dêr lêst fan.

Hè, en dy klachten wolle jo kwyt en as dy klachten der net mear binne, hâldt ek yn dat jo lichem sûner is. En mei in sûner lichem hâlde je it natuerlik langer út.

Hè, dus it is in bytsje sykjen tink ik en miskien ek bekomme fan de skok dat jo no opiens in chronische sykte ha. Uh, fan ja, wat hâldt it foar my yn en ja, wat wol ik wol ynleverje oan wat ik no ha en wat wol ik per se net kwyt. No ja, dat is sykjen en dan ek even sjen wat dan it effekt is op de kwaliteit fan de, fan de klachten.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

Ja, en hoe sjocht it ferfolch der no út? Moat ik noch nei it sikehûs? Moat ik nei jo of nei de húsarts?
Ja, nee, yn prinsipe sille je mei type twa ûnder kontrôle by de húsarts bliuwe. Hè, jo binne no by it sikehûs west omdat se dêr de diagnoaze stelle. By type twa is it meastal sa dat je by de praktykûndersteuner telâne komme. Hè, de húsarts hat in praktykûndersteuner op ferskate mêden en der is ek ien dy't foar diabetes is. No, en dy, dêr sille je regelmatich in ôfspraak mei ha, dat sil yn ieder gefal ien kear yn 't healjier wêze.

Uh, en dy sil dan ek de sûker even kontrolearje en miskien moatte jo fan te foarren ek even in oantal dagen byhâlde hoe't de bloedsûkers, hoe heech dy binne. En dan kinne sy ek noch sizze fan it giet de goede kant út of net.
En hoe mjit ik dat dan?

Freestyle libre, sorry, ja.

Ja. Uh, dat is in hiel lyts, in rûntsje sis mar. Uh, en dat wurdt mei in applikator, neame se dat, hâldst tsjin de earm oan, meastal sit er oan 'e ûnderkant fan 'e earm, dy wurdt deryn sketten mei in nuddeltsje sis mar. It nuddeltsje giet der wer út, en dan bliuwt der in hiel tin triedsje sitten en dy mjit sis mar de bloedsûkers. No, as jo dy krije kinne, moatte we even, wol ik wol even foar jo achteroan om te freegjen oft dat kin. Dan kinne jo, ja, foar it iten en nei it iten sjen fan wat docht myn bloedsûker. En faak wol sa'n praktykûndersteuner fan 'e húsarts, dy wol fan te foaren even witte fan de ôfrûne trije dagen, fan wat ha jo iten.

Ja, no ja. Dat soe op sich wol kinne.
Hè, en ek dêr wol ik noch bêst in kear, hè, op in oare kear noch in kear wer weromkomme, om dêroer te praten, hè, want bloedsûkers is natuerlik wol in hiel apart ferhaal. En echt wol in protte ynformaasje miskien ek.

Hè, mar dat we dan sjogge fan wat binne no, tusken heakjes, normale bloedsûkers en hoe heech soene se wêze moatte nei it iten en al dat soart saken. Hè, mar it kin ek wêze dat dy net fergoede wurdt en dat jo dat mei jo finger even in prikje dwaan moatte, mar ja, dat uh, dat doar ik no net te sizzen, want dat hinget in bytsje ek fan de fersekering ôf. Ja.
No, tankewol foar alle ynformaasje.

Uh, ik kin bijvoorbeeld oer in wike of oer twa wike, soe ik wer weromkomme kinne, om noch in kear te sjen fan hé, watfoar fragen binne der noch? Of binne der nije fragen by kaam bijvoorbeeld.

No, om dan even te sjen fan ja, hoe gean we dêrmei fierder. Hè, want dan ha jo ek fjirtjin dagen dit medisyn hân, jo ha aanst neitocht oer hè, it iten en oer it bewegen. Jo ha it miskien mei jo partner der in kear oer hân of in pear kear oer hân. No, en dan ris even sjen, wat wolle je dan noch? En ik sil dan yn ieder gefal by de húsarts in ferwizing foar de diëtist oanfreegje, mar dat kinne jo sels ek dwaan as jo wolle. Dus dat jo de húsarts belje en sizze fan goh, hè, kinne jo my trochferwize nei de diëtiste?

Ja. Moai, helder. Gean we mei oan 'e slach.
Ja? Ik lit in kaartsje achter mei myn telefoannûmer dus as der noch wat is, dan kinne jo altyd even skilje en dan sjoch ik jo oer fjirtjin dagen wer werom.
Ja, tankewol.